Wêr kin ik dy mei helpe?
No, ik ha no de lêste pear wiken in bytsje lêst fan dat ik minder hear. Uh, as ik yn 'e auto sit, dan moat ik it lûd fan 'e muzyk wat hurder dwaan om in bytsje itselde te hearren. Ik kin minsken wat minder ferstean. Uh, it fielt in bytsje asof der wat druk op 'e earen sit, dus in bytsje in sûzend gelûd soms. Uh, en foarnaamlik oan it rjochterear. Uh, it fielt ek wat fol, asof der wat earsmar yn sit. Uh, ja, en soms docht it ek in bytsje sear oan de rjochterkant, mar dat is pas sinds in pear dagen sa. Uh, en ik krij der soms ek wat pineholle fan.

En it is sinds in pear wiken seist?

Ja, stadichoan wat mear. Uh, no, oan it begjin merkst it net hielendal natuerlik, dan is it wat, wat minder. Uh, mar de ôfrûne dagen merk ik wol dat it wat minder wurdt, dat ik steeds minder hear en dat it ek wat sear docht.
En it is ien ear, dyn rjochterear seidest?
Uh, ja, foarnaamlik it rjochterear, ja.
Oké. En hearst der noch wol wat mei?
Ja, dat wol.

Uh, nee, net earder.
Oké. Bist ferkâlden west? Koartlyn of no noch?
Ja, in bytsje.

Ja, dat wol.
No, sil ik earst even sjen yn 'e earen. Dan sjoch ik earst even yn it, no, goeie ear, even yn dyn linkerear. Uh, dan sjoch ik der even yn. No, dat is fierder skjin, hè, ik sjoch der even yn ter fergeliking eigentlik, hè, want elk ear sjocht der soms wat oars út, dus dan kin ik even fergelykje hoe't it by dy in normaal ear derút sjocht. En dan kin ik even fergelykje mei no dat rjochterear, hè, dat no klachten jout. No, sjoch ik even yn dyn rjochterear. Ja, dêr sit inderdaad wol earsmar yn. Uh, no, it liket my goed om dat even út te spuitsjen. Hast oait yn it ferline uh, middenoorontstekingen hân of oare klachten mei de earen?

Oké. No, dan gean ik it even útspielen, dat doch ik mei waarm wetter. Uh, gewoan in grutte spuit fol mei waarm wetter, dan spuitsje ik der wetter yn en dan hâldsto in bakje derûnder en dêrmei fange we dat wetter wer op en hooplik komt de prop der dan mei út. Uh, no, dan, hè, mocht it no, hè, as ik begjin, ik begjin foarsichtich oan. Uh, stel, it is sa dat it hiel bot sear docht of do wurdst wat dûzelich bijvoorbeeld, dan moatst it even tsjin my sizze. Ja?

No, sil ik begjinne?

Is goed. No, hjir komt it hear. We gean rêstichoan. Ja. No, der komt al in bytsje út, mar ik tink net dat it alles is, dus ik moat noch even in kear spuitsje. Ja, no, dêr komt er der al moai mei út. Sil ik even kontrolearje oft it helemaal fuort is. Bist net duzelich of yts dergelijks?

Nee? Oké.

No, sjoch ik der even yn. No, ik sjoch wol, it is wol in bytsje read, it trommelflues sjocht der fierder goed út. Sit gjin gatsje of yts dergelijks yn. Uh, it is wol in bytsje read inderdaad en dat komt wierskynlik omdat dy prop dêr sitten hat. Hè, dy sit dêr dan te broeien, dan kin dat net no goed opdrûgje yn it ear. Dus dan hast faak dat der wat irritaasje ûntstiet. No't it derút is, dan oer it algemien herstelt dat fansels wer binnen in pear dagen. Mocht it no sa wêze datst pine hâldst of datst bijvoorbeeld hiel bot jokte hast of dat der rommel útkomt, ja, dan moatst wer even belje yn ieder gefal. Stel dat it sa is datst asnoch it idee hast datst minder hearst, dan kinst eventueel miskien in kear even in pear dagen noasspray besykje, want it kin wêze dat de buis fan Eustachius wat tichtsit oan dy kant. Hè, dat is it buiske, dat rint tusken it midden, tusken it middenear en dat komt út achter yn 'e kiel, noas, bytsje dy oergong. En dy soarget derfoar dat de druk achter it trommelflues itselde is as de bûtenlucht. En as it buiske tichtsit, ja, dan krijst, kinst in oerdruk of in ûnderdruk krije achter it trommelflues. Ja, dan komt der echt druk, hè, dan kin it net mear goed trommelje sis mar, it trommelflues, dus dan kinst ek wat pineholle fan krije soms en wat dûzelichheid, earsûzjen. En dy spray, dy kin der soms foar soargje dat dat buiske dan wer iepengiet. Hè. Hè, moatst gewoan yn dyn noas spraye uiteraard en dat komt wol achter yn 'e noas en dan soarget dat derfoar dat dat slijmvlies dêr wat slinkt en dat dat buiske miskien wer iepengiet. Dy. Dy spray, dy meist net langer as in wike achter elkoar brûke.
Dat is fan dy sterke mentholspray?

Mar meastal is it nei in pear dagen, as it nei in pear dagen noch niks dien hat, dan kinst der ek wol mei stopje, want dan hat it ek gjin effekt. Ja?

En oars, dan kinst eventueel noch wer belje en dan in ôfspraak meitsje by de húsarts.

Nee, yn prinsipe earst net. Uh, it is yn prinsipe earst ôfwachtsje. It kin bêst wol wer ris weromkomme, uh, it is natuerlik no in kear ûntstien. Want noch wol even belangryk om te witten, hasto wattestaafkes of yts dergelijks brûkt?
Ja, ik ha wol mei wattestaafkes probearre om it der wat út te heljen.

En dat die wol wat, mar op koarte termyn, ja, it helpt net, in pear oeren letter wie it der wer.
No ja, goed, wattestaafkes, dat advisearje we inderdaad júst net om te brûken. Want wattestaafke, it watsje op sich is faak even dik as dat de gehoargong breed is, dus eigentlik, ja, dan sjochst wol dat der wat earsmar oan sit, mar eigentlik triuwst it der dan júst fierder yn. Hè, do komst der net omhinne datst it mei in skepbeweging derút krije kinst ofsa, dus faak triuwst it der júst yn. Hè, en dan krijst júst faak makliker in ophoping fan earsmar yn it ear. Ja, en dan kin it eigentlik dit soart problemen júst oan stean. It kin dus wolris wêze dat it, dat it toch noch wer opnij ûntstiet, ûndanks datst gjin wattestaafkes mear brûkst. Dat hat soms te meitsjen mei, ja, dat de produksje fan it earsmar wat omheech gien is en miskien de ôffier dêrfan net mear helemaal goed rint. Uh, ja, dêr kinst eigentlik net hiel folle oan dwaan. Uh, as dat wol hiel snel wer weromkomt en moatst echt faak wer weromkomme, advisearje we wolris om bijvoorbeeld moarns oalje deryn te dwaan en dan jûns even flink de dûskop derop te hâlden. Hè, soms komt de rommel der dan wat makliker mei út, hè, dat earsmar is echt in fette substânsje en dat kin wat yndrûgje en dan giet dat der ek lêstiger út en dy oalje soarget der dan foar dat it mear maklik derút te krijen is.

Mar ja, soms is it net afdoende om dat sels te dwaan, hè, mei de oalje. En ik soe it ek net hiel faak dwaan, it is heechút ien kear yn 'e twa wiken ofsa datst dat dan ris dwaan kinst. Hè, it is net de bedoeling om dy earen, hè, dy hiele gehoargong echt hiel fochtich te meitsjen, dat is ek wer in voedingsbodem foar baktearjen en gisten om sich dêryn, ja, te nesteljen. Hè, dêr kinst júst wer klachten fan krije.
Ja. En kin ik dat spielen ek sels dwaan?
No, dat sei ik, hè, eventueel moarns dan in dripke oalje deryn om dat earsmar dat der miskien sit wat tinner te meitsjen, en dan jûns even flink dy dûskop derop en dat net faker dan ien kear yn 'e twa wiken te dwaan.
Oké. Dus net sels mei in spuit deryn?
Ja, do hast wol by de drogist inderdaad fan dy middeltsjes inderdaad, dy kinst deryn spuitsje. Ja, do kinst it besykje, mar ik ha toch wol faak minsken dy't sizze fan dat ha ik wol besocht, mar it hat my net genôch holpen, ik krij toch wer proppen deryn, dus. Mar kinst it besykje eventueel. Mar ik soe dat net, ek net hiel faak dwaan, want dat is echt itselde ferhaal, want dan hâldst elke, hè, moatst net te faak dy gehoargong hiel fochtich meitsje. Hè, want dat is ek, ja, dat is net oan te rieden want dan hast júst eigentlik, hè, datst sneller klachten krijst dêrfan. Ja.
En ik ha der no al in tiidsje mei omrûn, in pear wiken, kin dat ek kwea? Dat it, dat it der al even sit sis mar.
Nee, yn prinsipe net, nee.
Dat makket niks út oft it der in dei of in wike sit?
Ja, it is, it is, it ferminderet dyn gehoar, dus dat is lêstich, en do kinst der klachten fan krije, hè, krekt watst seidest, earsûzjen, hè, it drukt natuerlik soms tsjin it trommelflues oan. No, dat kin ek ferfelend wêze. Hè, dus soms kin dat wat pine jaan, it kin wat trochlûke inderdaad, hè, nei de holle of achter it ear sis mar. Soms wat nei de kiel ta sels. Hè, dus dat kin dy klachten wol feroarsaakje inderdaad, dus ja, op in gegeven momint komme minsken toch wol omdat it dan ferfelend wurdt. En faak hast de prop al langer, mar soms is it dan sa ast swimmen giest bijvoorbeeld, dan wurdt it wiid en dan kin sa'n prop ferskowe en dan leit er yn ien kear tsjin it trommelflues oan.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

Hè, ha minsken it oan beide kanten, ja.
En dat, dus dat, dat bytsje piipjende, sûzjende gelûd, dat is net hiel raar ofsa dat ik dat ha?
No, dat kin derfan komme, mar it kin ek in oare oarsaak ha. Soms is it net altyd dúdlik wêrtroch't it komt. Uh, ast dat no noch steeds hâldst, ûndanks dat dy prop derút is, ja, dan moatst miskien opnij eefkes belje en dan moatst miskien even by de húsarts oan, dat dy der even nei sjocht. Uh, foar de takomst is it sa, want ik frege der yn it begjin efkes nei, hè, as it, ast plotseling gehoarferlies hast, ja, dan moatst wol ek lyk belje. Dus no hast it, it giet langsumoan, hè, dy prop dy bout sich langsum op en op in gegeven momint hearst steeds wat minder. Faak is it de minsken op dy hinne, dy't dan sizze fan hé, wat hast de telefyzje lûd stean ofsa, hè, by wize fan. Uh, mar goed, as it yn ien kear eigentlik binnen in pear oeren, datst tinkst fan hé, ik ha yn ien kear, no, minder gehoar. Ja, dan is it wol yts datst wol echt lyk de húsarts bellest, want dat kin in oare oarsaak ha en dat is wol belangryk dat der goed nei sjoen wurdt. Ja? Hast noch fierder noch fragen oan my?
Dat wie it wol.

No, dan goeiedei fierder.